No, goeiemiddei.

En uh, ik moat der wol even yn komme hear.

Ja.
Fia de húsarts.
Ja, en jo hiene it befolkingsûndersyk mei allinnich in endoscopie.

Nee, dat kloppet, ja.
Hiene jo dat oan sjen kommen?
Nee, dêr bin ik wol wat fan skrokken, ja. Ja. It oerfoel my wol in bytsje moat ik sizze, want ik hie net in hiel soad klachten. Net mear as earder sis mar.
Nee. Jo hiene altyd al wol wat lêst fan de darmen?
Ja, altyd wol wat in, ja, moast altyd wol in bytsje oppasse mei iten en uh, no ja, mar ja, dat heart der tsjintwurdich ek hast wol in bytsje by. Ik hear teminsten allegear minsken dy't altyd wol wat oan klachten ha en in bytsje om it iten tinke moatte, net te skerp en net te sâlt en dit en dat. En ik besykje altyd wol sûn te iten, dus in soad fruit en griente en dan tinke je no, dit sil my net oerkomme.

En dêrom die ik ek gewoan mei oan dat befolkingsûndersyk.

Ja, it wie ek alle kearen earder wie it goed.

Dêrom bin ik wol in bytsje skrokken.

Fijn dat jim tegearre.
No ja, sjoch, twa witte mear as ien. En dy kin dan even wat dingen opskriuwe, hè, dan kin ik, hè, as we der net út komme of dat it my al in bytsje tefolle wurdt, dan, ja, dan kin dy my eventsjes stypje.
Ja. No, uh, der komt in soad ynformaasje op jo ôf en we gean dat rêstich ris even trochnimmen. Der is ek romte foar fragen, mar we sjogge even hoe't dat uh. Ha jo op dit momint al in hiele prangende fraach, dy't jo earst stelle wolle?
No, no ja, gean ik deroan dea, hè? Of net? Dat wol ik wol graach witte, mar ik hie al even wat socht op ynternet en ja, doe sei myn partner ek fan doch dat no mar net.

Want dan sjocht alles der sa min út.

No ja, dus dêr bin ik ek mar wer mei opholden. Ik tink, alle situaasjes binne ek wer ferskillend, dus miskien is it by my krekt even wat geunstiger as by in oar.
Ja. We ha sjoen dat der in tumor sit yn 'e dikke darm fan fjouwer sintimeter.

Dat is wol in hiel grutten, hè. Dat ik dêr dan gjin lêst fan hân ha.
Nee, nee.
Dat is wol apart.
Kin der allegear by langs, ja, wat je sizze, ik ha altyd al in bytsje lêst fan myn darmen. Dan is dat miskien ek net opfallen en dêr is dat befolkingsûndersyk wol hiel goed foar.

En dy, dy fangt alles sis mar. Hè, sa'n tumor ek, komt altyd in bytsje bloed ôf en dêrtroch kinne se sjen dat dêr wat, wat spilet en seagen se toch wol in ôfwiking.

Hè, en dêr ha se in biopt fan nommen.
Ja. Ja, dat wie net sa'n noflik ûndersyk fûn ik, mar ja.
Nee, nee. Nee.

Dêrtroch witte we no wol welke tumorsoart uh, it is.
Oh, der binne allegear soarten?
Ja, ja. Hè, en we ha sjoen mei de foto, hè, binne jo noch foar west, foar de longfoto. En foar de petscan binne jo west.
Oh ja. Ja, kloppet, ja.
Ja, en dêr sjogge we gelokkich dat der gjin útsaaïngen binne te sjen.
No, dat is al in opluchting, hè, dat skeelt.
En dat makket it plaatsje wol in stik geunstiger foar jo.
Geunstiger, ja.

It is net sa dat elkenien mei kanker oan 'e terms fuortendaliks ôfskreaun is?

In gruttere kâns, ja.

Ja, jo moatte operearre wurde inderdaad.

Uh, der wurdt in stik darm úthelle en de operaasje, kijkoperaasje is dat, en dan wurdt dat stik darm opstjoerd foar ûndersyk.
Mar wat hâldt dat yn dan, sa'n kijkoperaasje? Dat is dat mar in hiel lyts sneetsje?

It oare gatsje mei de, ja, dêr gean se snijen. It wurdt faak fia de robot dien op it momint. Hè, dus de sjirurch dy sit yn 'e robot te operearjen.

Wêrtroch't it noch nauwkeuriger gebeure kin.
Oh, en sa'n, en hoe stel ik my dat foar? Sit hy dan in pear meter fan my ôf ofsa?
Ja, ja. Kloppet, ja.
Dit is wol heal, healwiis.
Ja, ja. Seker.
Om te betinken dat der in operaasje is, ja, dan kinst fan ôfstân sis mar, ja.
Ja. Dat wurdt steedst, ja.
Ja, mar dat wurket wol goed? Dat is wol betrouber?

Dus uh, hè, dan krije jo in oantal gatsjes yn 'e búk en dan wurdt der in stik darm fuorthelle. Ik sil jo straks even in tekening meitsje, dan lit ik jo even sjen welk stik fan 'e darm sit.

Dat kloppet, der binne allegear lymfeklieren om de darm hinne.

Tsjong, en dat kinne je wol misse?
Dat kinne je wol misse, ja, seker. Ja. Hè, de darm is lang genôch en dit is, ik moat toch mar even in foarbyldsje nimme, it sit yn it sigmoïd sa't we dat neame en sa't jo hjir op dit plaatsje sjogge, is dat it S-foarmige diel fan de darm. En dat, hè, hjir sit de tumor en dit stik wurdt dan fuorthelle. En as jo dat ferlykje mei dizze hiele darm, dan bliuwt der echt noch wol in soad.
Ja, en fernimme je dat dan letter ek? As it sis mar, hè, it moat earst in bytsje wer opknappe, mar nei in pear wike, fernimst der dan neat mear fan sis mar?

Uh, en der binne miskien ek wol wat medisinen noch om dat wol wer op gong te krijen, hè, sa'n operaasje soarget derfoar dat it wol even stilstean kin. Mar dêrnei, no, moatte jo dêr eigentlik niks mear fan merke.

No ja, dat klinkt net hiel ûngeunstich, hè.

Ja, dat wurdt wol natuerlik ûndersocht, ja.
Ja. En dan sjogge we oft we ek alles fuorthelje kinne. Uh, en afhankelijk dêrfan uh, sjogge we oft jo noch gemoterapy of radioterapy nedich ha.
Dus der is ek in kâns dat dat hielendal net hoecht.
Ja, seker, ja.
No, dat soe wol hiel fijn wêze, hè. Gean we miskien dêr earst mar in bytsje op fokusje.

Ja, no, dat is wol moai. Mar hoe lang duorret soks dan? Foardat ik oproppen wurd foar in operaasje?
No, we skatte yn dat dat sa'n trije tot fjouwer wiken duorret.
Oh, dat fyn ik wol lang.
Ja, ja, snap ik, ja.
Hè, as jo witte dat der in soart fan tiidbom yn je liif sit, dan wolle je fansels wol graach sa gau mooglik.

Nee, dat begryp ik. Ja.
Ja, dus dat kin it prima hawwe. Hè, as it net koe, dan hiene we wol sneller

Ja, ja. Nee, dit kin prima.

No, dan fertrou ik dêr mar op.

Uh, jo komme noch even langs de ferpleechkundige om alles goed te besprekken. Hè, dy fertelt jo ek noch it ien en it oar. Jo komme noch langs de sjirurch, hè, dy giet de operaasje noch mei jo trochnimmen, dy kin mei dy robot dan ek noch wer
Ja, dat is it mei dy, dy kinne je dan ek even sjen miskien.
Ja, ja. En dan ha jim it der noch even oer hoe't dy opname der fierder út komt te sjen. Hè, jo moatte noch even langs de apoteek, it medicatiespreekuur.
Ja, want? Wêr is dat dan foar?
Hè, ik wit net oft jo medisinen brûke?
Nee, ik brûk hielendal neat.
Nee, no, hartstikke moai.

Mar ja, dat witte se wol toch? Want it is in pasjintedossier.
Folgens my wiene jo noch net bekend hjir yn it sikehûs.
Nee? Oh. No ja, ik ha hjir wolris west, dus dan tocht ik.

Hè, dus dy kin dan ek gelyk útlizze hoe't je narkoaze, want jo gean ûnder narkoaze
Dus it is wol ûnder narkoaze, it kin net mei in pleatslike. Oh. Dus it is wol in gruttere yngryp as.

No, ik tink fjouwer lytse prikjes, dat stelt ek net safolle foar, mar.
Nee, mar je binne toch gau twa oerkes wol beuzich.

Dat is wol lang, ja.
En helemaal mei dy robot, dat duorret soms krekt wat langer.
Is dat sa? Ik tocht dat in robot it wurk út hannen nimme soe.
Ja, dat soe maklik wêze, ja. Nee, dat wurket, hè, want dat is echt presyzjewurk dus uh, duorret it wat langer.

Uh, no, tidens de operaasje binne de risiko's binne der dat der noch ûntlêsting yn 'e búk komt. Uh.
En meist ek net mear ite seker dan.
Je meie twa oeren fan te foarren noch wat drinke. En seis oeren fan te foarren noch ite.

Dus it leit der even oan hoe let de operaasje is.
Ja, en dan kinne je it bêste mar moarns operearre wurde, want dan.
Ja, hoege je net sa lang nuchter.

Nee, nee.

Uh, en dan uh, ja, de measte minsken bliuwe wol twa nachtjes dêrnei.
Twa nachten, oké.
Ja. Minimaal. Der binne hiele flotten, dy gean de folgjende dei al nei hûs.

En sommigen moatte toch krekt wat langer bliuwe
Wêr hinget dat dan fan ôf?

Hè, dat binne wol foarwaarden. Jo hoege der net drekst ûntlêsting fan te hawwen, mar de darmen moatte al wol wat oan it wurk wêze om wer nei hûs ta te gean.

No, dat is yn prinsipe te dwaan mei de parasetamol.
Want sjoch, se helje der wat út, mar it moat ek wer oan elkoar tink.
Ja, seker.

Der heart wol wat pine by sis mar. Mar oer it algemien is it goed te dwaan mei de parasetamol en we jouwe der faak ek noch, no, in NSAID, yts fan diclofenac is dat.

kin wêze dat dat krekt wat oars is.

Mar hiel faak is dat ek net nedich.
Nee, no.
Dat is hiel wikseljend. Mar jou foaral goed oan hoe't jo jo fiele.
Ja. Mar yn teory soest nei twa wike hast wol wer oan it wurk kinne sis mar?
Dat leit deroan watfoar wurk oft jo ha?
Ja, burowurk doch ik, ja.

It is net hiel swier lichaamlik wurk.
Nee.

Dan klinkt twa wike wol frij flot.
Ja, oké. Dus ik kin better mar fan in moanne útgean.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

Ja. Dat moat ik yn it foar dan noch mar even dwaan miskien.
Ja, ja, of wat help miskien derby freegje.

Jo man wat ekstra oan it wurk sette.
Ja, kin ek ja. Bêst, ja.
Hoe klinkt dat allegear?
No, ik moat it noch even ferwurkje, ja. Mar it falt my net ôf neffens wat ik op ynternet sjoen hie, tink ik no ja, dit is miskien net de alderdreechste foarm. Mar ja, je witte net goed, ja, hoe't it aanst, as ik aanst thús bin, dan ha ik miskien wer in hiel soad fragen, hè. Hoe wie dit en hoe wie dat en uh, ja.
Ja, ik soe ek.
Mar ik tink no fan ja, ik begryp wol ûngefear wat der no uh, komme sil. En wat my te wachtsjen stiet. En dat is wol, no, moai yn fazen fan earst dit en dan dat en dan dat en dan, no, fjouwer oant seis wiken kalm oan, no ja, dêr sjoch ik ek wol in bytsje nei út trouwens.

Yn it geunstichste gefal, ja.
Ja, mar is it dan ek, ha je dan ek mear kâns om it dan wer te krijen?

Of hoecht dat, is it hielendal?
Dat hinget dus even fan dy weefsel, dat weefselûndersyk ôf.

Hè, mar as dat der allegear út is, dan ha jo likefolle kâns as in oar om it te krijen.
Ja. Mar hoe komme je hjir no oan dan?

Hè, krekt as roke of in soad read fleis ite, uh, overgewicht, dat binne in oantal fan dy foarbylden. It kin familiêr wêze.
Oh ja. Mar as dat it is, dan ha jo wol kâns dat it wer komt miskien. As it erflik is.
Ja. Der binne, ja, bepaalde syndromen dy't je ha kinne, dan soene we dêr ûndersyk nei dwaan moatte.

Want wat wie jo leeftiid ek alwer?
Uh, fyftich.
Fyftich. Ja. Ik wit even net út 'e holle wat de leeftiidsgrins is, mar by de, hè, by hiele jonge minsken, hè, dy't rûn de tritich jier binne bijvoorbeeld, dy't it no krije, dan is it wol opfallend omdat dy it oer it algemien net krije. Uh, en dan dogge we wol faak ûndersyk om te sjen fan is der, no.

In syndroom wat je ha.

Nee. No, nee, mar dan soe it, no, jim meie, no ja, dan moat ik my mar in bytsje foar eagen hâlde dat it uh, in operaasje is en dat it nei in pear moanne eins wer foarby wêze kin en dan bin ik wer gewoan sûn, lykas elkenien en as hjirfoar.
Ja. Jo ha natuerlik wol in operaasje hân, dus dat
Ja, moatte je net ûnderskatte miskien, nee.

En moat je no ek medisinen brûke altyd, letter noch? Of is dat allinnich dy pynstillers nei de operaasje en dêrnei net wer?
Nee, dy pynstillers kinne je nei de operaasje wer ôfbouwe. Uh, we skriuwe no ek wolris movicolon foar en dat is in poederke foar de ûntlêsting, om dat wat op gong te krijen. Uh, ûntlêsting kin wolris wat wikseljend wêze, mar dat is, dat is, moatte je sjen hoe't dat giet. As jo dat no ek al wolris
No, dan kinne we miskien noch in ôfspraak mei in diëtiste meitsje ofsa, om dat ris te besjen.
Ja, dat is noait ferkeard om te sjen fan hoe is jo fiedingspatroan op it momint en uh, hè, goed eiwiten ite is belangryk foar it herstel.

Hè, dêr sille we tidens de opname ek goed nei sjen.
Ja, moai. No ja, ik tink dat ik mar gewoan net fierder sjen moat as dy seis wike earst en dan derfan útgean dat it allegear in bytsje tafalle sil. En dan ja, as it net sa is, dan kinne je dan altyd wol wer yn panyk reitsje miskien.

Ja, dat kin wolris even in teloarstelling dan wêze

Dêr wurde je faak net better fan, hè? Twa kear achter elkoar.

Mar lit it foaral even op je ynwurkje en wat je sizze, der komme noch wat fragen, skriuw se op. Jo komme noch langs de sjirurch en langs de ferpleechkundige, dêr ha je noch in soad romte om fragen ek te stellen.
Ja, mar ja, dat is dan oer trije wike ofsa miskien, mar as ik no uh, no, sis mar oare wike tink fan ja, mar no begryp ik it hielendal net mear, kin ik dan ek noch even ien belje? Of moat ik dan by de húsarts wêze ofsa? Of kin ik dan jo wer belje of hoe?
Uh, no, ik soe inderdaad even sjen wannear't dy ôfspraak stiet, hè, mei de ferpleechkundige wêr't jo komme, dat is eigentlik ek in bytsje jo fêste oansprekpunt gedurende dit trajekt.

Dus dan, ik sil even in kaartsje meijaan, mei de
Ja, nee, mar fan no ja, stel, dat ik no dit fertel yn 'e hiele famylje en dan hear ik ynienen dat wit ik it hoefolle yn 'e famylje dit ek hân ha, ja, dan tink ik oh blinder, dan is it miskien wol erflik ofsa. Ja, en dan wol ik wol eventsjes miskien eventsjes kontakt ha ofsa.
Dan meie je altyd even belje.
Ja, as ik der net fan sliepe kin ofsa.

Wy stelle jo húsarts ek op 'e hichte.

Fan uh, we ha dy wit der ek fan.
Ja, dat is ek wol moai.

Ja, in hiele bêste, bêste frou is dat.

Hè, dus dan kinne je dêr yn prinsipe ek altyd uh, terjochte.
Ja, dat is wier. Ja. No, dan wit ik sa wol genôch tink ik. No, do noch fragen? Nee, ek net? Oké. No, dan tink ik dat we sa mar even ôfskied nimme moatte.

Ja, goed. Tot dan.